No, goeiemiddei. Dêr wiene je wêr even. En hoe giet it mei jo?

fertel, wêr ha jo lêst fan?
Uh, no, ik bin de lêste tiid wat ferjitachtich. De hiele tiid helje ik dingen troch elkoar en ik, ik bin even, ja, ik bin gewoan yn 'e war.
It paad in bytsje bjuster?
Ja. Ik wit it allegear net sa goed mear.

No, ik, ja, ik hie lêsten by de kassa, ik woe bôle ôfrekkenje, ja, toen wist ik yn ien kear net mear wat myn pinkoade wie. Dus ja, toen bin ik mar nei hûs ta gien. Mar ik koe der net mear op komme, thús stie it natuerlik yn it kastke, koe ik it wol wer sjen, mar ik wie it spontaan ferjitten.
Ach. En ha jo dy mominten faker?
Ja, ek lêsten mei it tafel ôfromjen, hie ik per ûngelok de bûter yn de vaatwasser goaid en de pannen yn 'e kuolkast. Ja, ik wit ek net hoe't ik it foar elkoar ha hân.
Nee, nee. En jo merke it dus mei de pinkoade en mei dingen op te romjen, en uh, bijvoorbeeld as jo slagget it dan om ien te beljen?

Stokken. Ik ha it gewoan neist myn tillefoan dellein sadat ik wit wat ik moat dwaan. En dan sjoch ik dêr nei nûmers dy't wol belje, dus dat kin gewoan.

Uh, ja, dat, dat wol noch wol, dat wol noch wol.
Meastentiids wol, oké.
Mar ik ha wol lêst fan dat ik, dan wit ik net mear welke dei it is yn 'e wike en ik wit dan soms ek net mear welke dei it dan moarn wurdt. Dan bin ik in bytsje yn 'e war en ik meitsje my der eigentlik wol wat soarger dêroer, dat ik, no, toch wol merk dat ik dêr wat lêst fan ha.

Nee, dat kloppet.
En de medikaasje nimme, sokke dingen, hoe giet dat?
Uh, ja, dat, ja, giet wol goed. Ik ferjit it no wolris af en toe, mar net, net altyd. Mar ja.
En komt uh, witte jo ek oft it yn 'e famylje ek uh, foarkomt? Dat it.

Ja, myn beide âlders dy hawwe op lette leeftiid Alzheimer krigen. Mar fierder wit ik neat.
Nee, binne jo dêr ek bang foar? Dat jo no ek dat Alzheimer krije?
Ja, mar ja, dêr tink ik no wol oan, dat ik dat miskien wol ha kin. Want ik ha ek wol, neist it ferjitten ek wol wat in bytsje lêst fan, uh, no, fan dat ik in bytsje stimmingswikselingen ha. Dan merk ik oan mysels dat ik yn ien kear hiel oars my fiel. En dat, as ik dan bezoek krij, dat ik der eigentlik helemaal gjin nocht yn ha, dus ik sykje it ek net mear op.

Nee, nee, dat leau ik wol.
Ja, oké. It is lêstiger om inisjativen te nimmen.

Ja. Uh, ja, as ik it sa wat hear, hè, ik ferjit de pinkoade, jo binne soms wat yn 'e war kwa wêr't jo it spul bewarje, is it wol, kin it wat passe by in dementieel byld, no. Tink ik.

Ja, it klinkt wat hurd, mar dat kin sa wêze, en dan ha jo meardere foarmen fan dat je, soms it heden noch wol witte en it ferleden, of it heden net mear, mar it ferleden komt dan bot oan bod en it kin ek in bytsje fluktuearje. En wat jo sizze fan myn stimming wurdt der minder fan, ik ha nergens nocht oan, ik ha der ek gjin ferlet fan. Hè, dat kin inderdaad passe by, by in demintsy. Uh, even sjen hear, uh, wat dan helpe kin, is struktuer hâlde fan, hè, fan jo dei. Dus op deselde dagen. Ja, in soart fan rûtine krije, mar ek dat jo toch ûnder de minsken bliuwe en uh, en yn beweging bliuwe. Hè, rinne jo wolris in blokje om?
Uh, no ja, ja, ik kin net sa hiel goed mear rinne. Dus uh.
Oh nee, dat sil wol. It wol net sa goed mear, hè?
Ja, ik, rinnen dat wol net helemaal goed, en ik, ik kin it eigentlik net, ik hear it net, ik sjoch net helemaal goed, dus as ik dan wol bewege, ja, dat giet soms wol wat lêstich. Mar ik wenje noch op mysels, mar kin ik no noch op mysels bliuwe wenjen?
Foarearst sil dat tink ik wol slagje, it is miskien wol fijn as we dêr wat mear thússoarch ynsette, hè, ek foar jo dagstructuur, om de dagen wat nei in fêste rûtine gean te litten, hè, dat we jo helpe mei jo medisinen, mar ek op gong helpe mei it waskjen en oanklaaien. Want hoe giet dat, it waskjen en oanklaaien?
Uh, no, dêr rêd ik mysels noch wol mei. Uh, ek al, ja, is it natuerlik wat lêstich mei ek al myn fysike klachten natuerlik. Mar fierder kom ik dêr noch wol wat út.
Ja. Hè, want ek dêr kinne we dan wat yn biede en de casemanager demintsy kinne we ynsette, dy giet mei jo nei de praktyske saken sjen.

Dêr soe in middel hiel koart, der binne bepaalde middelen dy't it in bytsje remme kinne, mar oer it algemien sjogge we net in hiel soad resultaten dêrmei. En hat it faak mear bywurkingen dan dat it in wurking ha kin.

Jo kinne dat wol probearje, mar oer it algemien, hè, dan sjogge we nei twa, trije moanne wer fan goh, helpt it wat? Helpt it neat, ja, dan kinne we der miskien ek wol better mei stopje.
Oké, dat moatte we oansjen dus.
Ja, we soene it wol probearje kinne.
Want, do hiest ek frege oft myn âlders ek lêst hiene fan uh, Alzheimer. Mar is it dan erflik?
It kin erflik wêze, mar ek sjoen jo leeftiid en jo ha ek diabetes, seine we krekt, hè, kin it ek wêze dat jo wat in faskulêre demintsy ha. Hè, trochdat de bloedfaten wat oantaast binne. It kin soms ek in wêze.

Uh, no.
No ja, dan is dat dúdlik.